Ja, goeiemoarn. No ja, uh, ik moat de lêste tiid in hiel protte prûste en ha ek reade en jokjende eagen, wol. Ja, dat is hiel, en dan sit myn noas hielendal fol.
Oh, dat is ferfelend.
Ja, ja, ja. En no ja, soms, dan giet it ek noch wol gepaard, dat it dan dus mei in bytsje wat jokket op 'e hûd.
Op 'e hûd, ja. Op de hiele hûd, of allinnich de hannen? Of

En ha jo dit wolris earder meimakke?
Ja, dit komt regelmatich foar, it is allinnich soms net te sizzen wannear oft it komt dan.
Nee, no, dat witte jo eigentlik net?

Yts fan sjampoo feroare? Of dûsspul?

Nee, dat allegear net. It kin wêze dat as ik dus gewoan op 'e bank sit, dan komt it ynienen jûns let, mar it kin ek wêze dat as ik inderdaad in stikje rûn ha, dat it dan ynienen opkomt, mar ja, it kin soms ek de kombinaasje wêze. Jokjende reage eagen en in protte prûste, mar it kin ek apart wêze.

Ja, ja.

Nee, dat net.
Nee. En jo sizze no, as ik bûten rin of samar, komt der yn 'e famylje ek heakoarts foar of allergyen?
Uh, der komt, der sit by in oantal famyljeleden is it wol dat dy astma hawwe of hân ha.
Ja. En ha jo wolris in tabletsje probearre of noasspray of ha jo wolris medisinen probearre?
Hiel faak drogisterijen Ja, en soms dan helpt it wol, dan helpt it net, of ja.

Ja, dat hinget elke kear in bytsje wat derfan ôf wa't ik dan wat ha, dus uh, mar ja. It komt meastal in bytsje wat as it der al is, dus ik bin ek benijd oft ik inderdaad ek yts dwaan kin om it foar te kommen en as ik inderdaad, wat ik dan dus ek dwaan kin om dy klachten dan earst gewoan te ferminderjen.
Ja. Want ha jo no ek lêst?
Nee, no net.

Dit falt mei. Dus dit is foar my net dat it erch is.

Dit is gewoan normaal, ja.
En witte jo noch oft jo as bern ek klachten hân ha fan piipjende ademhaling of ekseemklachten?
Ekseemklachten wol as bern zijnde, ja.
En ha jo dêr dan ek hormoansalve foar hân toen? Of wettersalve? Brûke jo der no noch wat foar?

Mar ja.
En ha jo froeger ek wolris in pufke brûke moatten as bern, foar de ademhaling?

Nee. Uh, en hè, as jo dan bûten binne, merke jo dat jo simmers mear lêst ha of yn it foarjier of yn it neijier?

Echt it hiele jier troch?

Nee. Binne jo wolris benaud dêrby? As jo dy klachten ha?
Nee, it is mear dat der dan in soart hoastje noch wat bykomt.

Oké. En binne dy slimen dan wyt of trochsichtich of grien of giel?
Meastal in bytsje gielachtich.
Ja. Dus net benaud, merke jo wolris dat de kiel opset mei sokke klachten? Of de lippen? It bliuwt echt by de eagen en de noas en de hannen?

Oké. En ha jo foar dy hannen ek wolris wat probearre? In salfke ofsa?
Wat net?

Dat fariearret fan inderdaad, as it hiel erch is tot dy hydrocortisonspul, en oars dan is it allegear wat, ja, uh, foar de drûge hannen of, no.
Ja, de vaseline, cetomacrogol.

Bepanthen, ja.

En helpt dat dan?
Ja, soms wol en soms net.

Ja, dat fariearret ek. Dêr sitte ek allegear keuzes yn. Soms dan is it dus inderdaad wat skilfers en soms is it inderdaad wat, dat der wat uh, bultsjes komme. En soms jokket it en soms jokket it net, dus it is echt, ja, der is eigentlik gjin peil op te lûken.

It is wol strontferfelend.
Ja, seker. Ja, dat snap ik. En dy, want ik ha noch wat fragen, dy jokte op de hannen, hinget dat ek samen mei de snotterichheid en de jokte oan de eagen, of stiet dat los fan elkoar?
It stiet los fan elkoar.
Ja. En ha jo ek in idee wannear oft dy jokjende hannen komme? Is dat as jo bijvoorbeeld al ôfwasken ha of yn it wetter sitten ha of yn 'e tún wurke ha, yn bepaalde struken snoeid?
Uh, ik brûk altiten hânskuon.
Ja, oké.
Dus dat is it net. Dus dat, dat makket it foar my ek in bytsje wat, ja, want ik wol graach wêr't dy klachten weikomme en wêr't it op tsjut, mar it is gewoan sa, no ja, faach en random dat ik echt tink sayts fan ja.
Ja. En binne jo bekend mei in allergy?
Yn de sin fan?

Nee, wol allergysk foar katten.
Sjippe. Oké, wol foar katten. Ja. En is dat toen test of is dat út erfaring bleken?
Ut erfaring.
No, dan woe ik jo no wol even ûndersykje. Wat ik even dwaan gean is de eagen ûndersykje. Dus dan meie jo wol even op de bank lizzen gean. Uh, no ja, wat ik sjoch, is wat triennende reade eagen. De pupilrefleksen, dy binne goed op it ljocht, ik skyn even in lampke yn jo eagen. Uh, ik sjoch dat it eachwyt in bytsje read is. Hè, dat kin wol duide op in allergyske conjunctivitis. Uh, en ja, fierder sjogge de eagen der moai út. Út. ik gean noch even oankleurjen mei wat oranje kleurstof, dat is puer. Dus dêr komt in dripke, in dripke spul. Meie jo de eagen even iependwaan, dan drip ik it der even yn. net te folle knipperje. En uh, dan sjoch ik even mei in blau lampke nei it hoarnflues. No, dat sjocht der ek allegear goed út. No, dan gean ik de noas noch even ûndersykje, want ik sjoch dat jo ek wat snotterje. Meie jo gewoan rjocht foarút sjen. No, dat sjocht der ek allegear goed út. Ik sjoch gjin swollingen, gjin polipen. Uh, it is moai doorgankelijk, dus dat sjocht der allegear goed út. Lústerje ik noch even nei de longen, meie jo even djip suchtsje mei de mûle iepen. No, wat ik hear, is eigentlik oer alle fjilden normaal ademgeruis. Uh, gjin bygelûden, gjin slym. Dan. Dan wol ik noch even yn jo mûle sjen, meie jo de mûle even iependwaan en dan meie jo even A sizze.

No, dat sjocht der ek goed út. Uh, en dan meie jo jo hannen noch even sjen litte, want dêr sitte ek wat plakken. No, wat ik sjoch is readheid, wat skilferjen. Ja, hjir en dêr in pear rôze-reade bulten, dat docht my tinken oan urticaria en dat oare liket toch wol wat ekseem. Dus jo krije foar de hannen in salfke fan my en jo krije mei dizze klachten fan my in tabletsje, in anty-allergytabletsje. Dat is antihistaminica. En dat soarget derfoar eigentlik dat dy allergyske reaksje, want it liket der wol op dat jo allergysk binne, in bytsje heakoartsachtige klachten. Dus dat dy antihistaminica, dy ûnderdrukt eigentlik de oanmaak fan dy antihistaminicum, want dat feroarsaket jo klachten. Dêr kinne jo in bytsje suffich fan wurde, dus it advys is om dat foar de nacht yn te nimmen. En ja, miskien sliepe jo der dan ek noch wat lekkerder op. En uh, hè, foar de eagen kin ik eachdruppels jaan, dat as jo allinnich lêst ha fan 'e eagen, dat jo dêrmei druppelje kinne. Dêr sit eigentlik datselde stofke yn. Yn. ek anty-allergy eachdruppels. uh, en. Uh, en in noasspray. En dat is. En dat is in noasspray mei uh, en in anty-allergyske reaksje en in ontstekingsremmende reaksje, dus dêr sitte ek corticosteroïden yn, in. En dy meie jo elke dei brûke.
En moat ik dit allegear dus gewoan brûke as ik dus gewoan de symptoamen ha, of moat it ek dus gewoan om it te foarkommen? Want kin ik it foarkomme?
Uh, it foarkommen, dan kinne we it bêste ûndersyk dwaan, dan kin ik jo it bêste, kin ik bloedprikke litte en screene op bijvoorbeeld voedingsmiddelen. Uh, op kattehier, hûnehier, graspollen. Hè, dan kinne we eigentlik ûndersykje oft jo ergens in allergyske reaksje op ûntwikkelje. want ja, ik ha eigentlik gjin oanlieding, jo sizze sels ek, ik ha gjin oanlieding, dus ja, wêr't it oan leit, dat kin ik no eigentlik net dúdlik sizze. Mar dan soene we ek sjen kinne nei huisstofmijt bijvoorbeeld. Uh, en it it handich as jo in dagboekje byhâlde, dat as jo de klachten ha, dat jo opskriuwe fan hé, wat ha ik dy dei dien? Wat ha ik brûkt? Wat ha ik iten? En dan kinne we ynsicht kreëarje. En it bêste is, by allergyske reaksjes, om datgene dat de allergyske reaksje net mear of te iten of yn 'e hûs te. Hè, dus dat, ek hiel koart sein, as jo allergysk binne foar katten, dan moatte jo gjin kat nimme, want dan mije je de klachten.

Ja, dan kinne jo it bêste dy medisinen brûke yn dat seizoen.

En ja, dêr binne noch gerspollen, beampollen. Der binne allegear soarten pollen en elke gerssoart bloeit ek wer op in oar momint, dus dat is ek eigentlik monitoarje fan wannear krij ik dy klachten. Uh, want dan kinne je inderdaad previntyf dat piltsje alfêst nimme, hè, en dy, as jo eachklachten krije, dy noasklachten, dan kinne jo dy noasspray en dy eachdruppels moai brûke.
Oké. Ja.
Dus ik tink dat it goed is dat we wat ûndersyk dwaan gean. As út dat bloed net safolle dúdlikheid komt, dan kin ik jo altyd noch nei de dermatolooch stjoere. Hè, de hûdarts of de allergolooch en dan soene sy ek noch fierder ûndersyk dwaan kinne. Dan kinne se better spesifisearje eigentlik noch fan no, wêr ha jo lêst fan? Hè, by de dermatolooch kinne se dan plaktest dwaan of smarre se op lytse stikjes hûd, smarre se bijvoorbeeld sjippe en no ja, wat se dêr allegear presys dogge wit ik net, mar dan kinne se it echt helemaal útdjipje en dan witte jo helemaal wat jo net brûke moatte.
No, foar no is it wol fijn om dan inderdaad wat te witten wêr't de klachten weikomme en dat we der wat oan dwaan kinne, dus dan wol ik graach noch even de eachpillen en foar de noas en inderdaad ek de salve.

No, dus dy hormoansalve, dy meie jo twa kear deis brûke en dat twa wiken lang en dan meie jo fierder ôfbouwe, dus de tredde wike meie jo ien kear per dei smarre en dan de fjirde wike om de dei en dan stopje. En dan jou ik ek noch in fette salve, in kuolsalve of in cetomacrogol en uh, dat meie jo ûnbeperkt smarre. Mar de erfaring leart dat twa kear per dei, dat dat eigentlik it meast haalbaar is omdat it hiele dikke, muoilik smarbere salve is.
De fette.

Ja. Dan skriuw ik no de resepten foar en dan meie jo fuortendalik nei de apoteek om de medisinen op te heljen.
Moai. No, dankewol!
Graach dien.